Moarn, dokter.
Goeiemorgen.
Ik bin net sa noflik. Sinds juster bin ik sa benaud.
Ja, ik sjoch it.
Ik bin echt net lekker.

Ik fyn it net noflik, dit is net goed sa.
Nee, nee, dat klinkt ek net goed. Dus uh, benaud en jo hoastje wat bloed op, hear ik. Hast fierder noch klachten?
Nou, it docht my sear op it boarst en it hert dat klopt. En no, ik bin der lang net goed fan.
Nee, nee. En ik sjoch ek, je binne wat bleek, sjoch ik.

En uh, sinds juster binne dizze klachten der?
Ja, ja. Juster, toen ynienen, toen, no, gatverdarrie, en it wurdt allinnich mar erger. Ik tink dat ik fannacht ek net sliept ha Dus ik tocht fan 'e moarn gelyk mar belje.
Ja, nee, hiel goed. En uh, ha jo bûten, hè, dat ik hear foaral klachten by de longen, dat it dêr sit, fierder noch oare klachten ergens oan it lichem? Of is it echt allinnich de koartademigheid en it net lekker wêzen?

Oké, ja. En ik sjoch dat jo no trije wike lyn operearre binne, oan de, oan de heup.

Ja, ik sit yn it revalidaasjeproses en dat uh, no, de fysio komt sa no en dan en ja, dat kostet even tiid mar dat giet wol goed.

Fierder gjin gedoe mei hân, gjin komplikaasjes en uh, dus nee, dat giet fierder goed.
Oké. Uh, no, ik gean even nei it hert en nei de longen lústerje. Dus meie je it shirt even omheech dwaan, dan kom ik mei de stetoskoop, dy kin wat kâld wêze. Even in pear kear djip suchte. Ja, ja, ik, hè, it hert dy hear ik moai. Gjin ôfwikingen. Hy giet wol wat hurd. Uh, ik hear wol wat uh, no, wat in muoiliker ademgeruis. Uh, hè, en ik wol graach fierder ûndersykje wêr't dat weikomme kin. Dat past ek wol in bytsje by dat jo sizze dat jo benaud binne en net goed ademhelje kinne, dat gefoel. Uh, dus ik woe even mei in fingerprikje in stofke yn it bloed prikke. Hè, ek omdat jo krekt operearre binne, uh, kin it wêze dat uh, der in bloedpropke ergens yn it lichem ûntstiet. Kin ek yn 'e longen en dan kin it wêze dat, hè, dat je benaud wurde en dat de gaswikseling muoiliker giet en mei dat stofke kinne we sjen oft der ergens in bloedpropke yn it lichem sit.
Dus dat soe dan toch fan dy operaasje komme kinne.

Oké. No, ik wol graach dat je my helpe want dit, sa kin it net.
Nee, nee, nee, dat snap ik. No, dan dogge we even in fingerprikje. Dan giet dy even yn 'e masine en dan komt dêr sa in útslach út. En uh, want nei dy operaasje, ha jo toen ek medisinen meikrigen foar it bloed ek?
Ja, ja, ik hie fan dy prikjes, dy moast ik sa lang, net te folle, no ja, dan de earste pear dagen ha ik net folle bewogen, moast ik dy prikjes dwaan, dan kaam de thússoarch even lâns, dy hie dat.

Oké. Ja, oké. Uh, no, ik sjoch hjir de útslach fan it stofke dat we prikt ha. Dy is wol echt oan 'e hege, dy is wol echt heech. Dus we gean, hè, ik tink dat der miskien in longemboly oanwêzich is. Dus ik gean no de spoed beljen, dan meie jo dêrhinne. En uh, dan gean se dêr even in foto meitsjen fan de longen en miskien noch in CT-scan om te sjen oft der propke sit en wêr't dy dan sit.

Uh, en dy soarget der dan foar dat it propke sich oplost en dat jo ek wat rommer ademhelje kinne.
Ja. En dat propke kin net fuortsjitte en dan ynienen noch ergens oars komme? Want dat fyn ik wol wat eng.
Ja, dat snap ik hiel goed, dat je dat eng fine. Uh, ja, uh, dat wolle we fansels net, dat dat gebeurt. Uh, ik sit te tinken, miskien kin it wol dat dat omheech sjit nei in hersenynfarkt, mar dat wit ik net seker.

Ik wit by boezemfibrillearjen kin it wol, mar.

Uh, even tinke, hear.

No ja, dus we moatte mar snel, datst yn it sikehûs komst, en dan soargje se dêr dat dy bloedfertinners starten wurde, en dat, ja, dat is wol in behanneling dy't even duorret. Earst yn it sikehûs, hè, dan wurdst ek monitord, en uh, dan kinst nei hûs mei of prikjes, of tabletten. En dat duorret wol sa'n trije maand, datst dêroan sitte moatst.
Dus ik moat no straks fuort troch.

No, dan moat ik even iemand freegje dy't derhinne moat, want moat ik ek spul meinimme, tinke je?

Ja, oké. No, as dit mar oergiet, dan bin ik al blij.
Ja, it is belangryk om, hè, ik snap dat it dreech is, mar om rêstich te bliuwen. Ik pak noch even in tankje mei wat soerstof, dan ha jo it miskien even wat makliker tidens de rit. En dan uh.
No, bêst. Tankewol.
Ja, sa mar.